Even sjen, ja. Dit is petear ien, tusken dielnimmers hûndertachtentweintich en twa. Ik soe sizze, gean los.
Ik hie in fraach eins oer myn foet, want ik ha no ik tink sûnt trije moannen uh ja lêst fan myn fuotten, en ja it is gewoan hiel erch pine. En ja, ik fiel it foaral wannear't ik wekker wurd en dan fielt it gewoan hiel stiif en dat dan hiel lang.
Ja en dat is dus no sinds in skoftke?

Oké, en wêrom bist no by de pedikuere kommen? Omdatst tinkst dat ik dy miskien dêryn ferwize kin? Nei in spesjalist, bijvoorbeeld?
Ja, ik wit net sa net goed wat it is, dus ik frege my ôf oftsto miskien witst wat it wêze kin, want ik ha noch noait echt earder sayts hân.
Oké, dan sille we even sjen. Dan sil ik earst ris even fiele oft it ek waarm is. No, inderdaad, de fuotten binne wol wat waarmer en echt in bytsje opset, wat ferdikt, sjoch ik. En dyn bewegingsapparaat, sa't we dat neame, de gewrichtjes lykje inderdaad wol in bytsje ûntstutsen. Ik tink datst miskien dochs even trochferwezen wurde moatst nei in reumatolooch en dat kin fia de húsarts. Dat kin ik net dwaan. Soe dat wat wêze?
Mar wat is reuma dan presys?
Mar meastal by âldere minsken, dus it is wol frappant datsto as sa jong al lêst dêrfan hast, dus ik soe dêr wol even fierder yn foarsjen as ik dy wie.
Ja. Want kin it oergean?
Yn prinsipe giet reuma noait wer oer, mar kinst it wol stagnearje of stillizze, troch, no ja, goede medisinen. Mar dat moat dus in reumatolooch beoardielje. En se kinne dus in scan meitsje. Der is fan alles wol oan te dwaan. Hoechst net te tinken fan no ha ik dit en no wurdt it allinnich mar slimmer, dat kinst hiel goed begeliede.
Oké. En kinne myn bern it ek krije, as ik it ha? 02:44 S: Reuma is net erflik.

Safier as we no witte.

Ja, dat kin dermei te krijen ha, omdat de ballast wat te folle is. Miskien ast wat te swier bist, dan soest wat oan dyn gewicht dwaan kinne, ast dat sels ek fynst en dan soest dêr miskien nei in diëtist ta gean kinne om dyn ytpatroan wat oan te passen. En no ja, ast sportst, dan soest dat miskien wat mear yn stikjes dwaan moatte. Net yn ien kear in grau oere of twa oeren achter mekoar, mar sizze fan ik gean in kertier sporte, ik gean kuierjen bijvoorbeeld, mei dy nordic walking stokken, dan brûkst alle spieren, ek fan 'e earms. Hè, dan smytst de earmtakken foarút en dan brûkst alles en ast dan wurch bist, dan giest sitten en dan giest it bijvoorbeeld middeis nochris even dwaan. En swimme is hiel goed.
Oké, ja. En ik ha hjir mei myn wurk ek in hiel soad lêst fan, want ik sit de hiele dei en dan gean myn gewrichten gewoan noch mear sear dwaan. Mar, ja, sil de pine ek minder wurde, mei goede begelieding?
Seker, dat is sa. Ja, dat kin wol. Mar it is inderdaad net goed as je in hiele dei sitte. Dat is better dat je sa no en dan ek ris even yn beweging binne. Dus miskien ek ris even stean, of miskien in heger buro, dêr't je by stean kinne, dat je net altyd sitte. Of in bytsje hinne en wer rinne kinne.
Dus ik kin wol gewoan rinne as ik pine fiel?
Ja, júst moatte je yn beweging. Mar je moatte it dus net te folle achter elkoar dwaan. Je moatte it yn stikjes hakke, dat je sizze fan ik doch hiele dagen, no en dan even gean ik yn beweging. Want rust roest. Hè, dat is net goed. Dus. Dus hoe mear oft bloedtrochstreamingen troch jo gewrichten komme, hoe mear oft ek fan dy ûntstekking ôffierd wurdt nei jo nieren, en dat pisje jo. Dus dat is allinnich mar goed. Goed ite, gesûn ite en sa't. En sa't wy it leard ha, net te folle read fleis en bargefleis, dat is wol bewezen dat dat net goed is, foaral net foar reumaminsken. Wêr't him dat yn sit, dat kin ik net sizze, mar dat blykt, dat dat de ûntstekking triggert. Triggert. net in frysk wurd foar. Dankjewol en dan sil ik mar even nei de húsdokter gean. Ja, dat is it bêste. En fierders, foar de fuotten, om in goede soarch te jaan, dat soe ik wol dwaan kinne om jo de rie te jaan yn 'e skoechkeuze. Hè, miskien wat ferlichting mei steunsoallen as it nedich wurdt yn 'e takomst, dat is allegear mooglik.
Oké.